Jo, wat ik lêzen ha, jo binne hjir kaam, jo hat wat uh, jo moatte faker plasse en jo binne hiel erch toarstich. Ha jo ek wat minder gefoel yn 'e foet en wat stekkende pine dêr? Kloppet dat allegear?
Ja, en ik, no ja, witst, ik sport normaal hiel folle, ik doch in soad oan bewegen. Fitness en dat soarte saken. Dat ha ik no net dien. Ik ha ek gjin dieet, mar ik bin toch ek noch kilo's kwyt. Ik fyn it net erch hear, ik bin der rouwich om. Mar toch, it liket my net hiel gesûn en dat yn kombinaasje, dat ik, no, ik ha it idee dat ik ek blaasûntstekking hân ha. En dat fyn ik ek net sa fijn, en ik drink wol in soad, mar ja.
Hoe wie de urine de ôfrûne tiid? Wie dat gewoan helder, of wie dat wat troebel? Of wie it wat readachtich?

Nee, mar dan sille we sawiesa eventsjes urine ôfnimme en dan kinne we dat sawiesa even opstjoere en sjen fan is der wat, of is der net wat. Dan kinne we dat ek gelyk útslute, mocht dat needsaaklik wêze. En even sjen, jo binne ek wat wurger de lêste tiid en jo sjogge ek wat minder sa, ha jo my ferteld.
Ja, ja, ik ha inderdaad wat mear myn bril op dan normaal. Dy ha ik eigentlik allinnich mar op mei it lêzen, mar ik, ja, ik sjoch noch wat slechter, ik tink no, ik ha krekt twa moanne lyn yts hân mei de bril en it is allegear wol goed, mar ik sjoch no sa wazich. Ik ha dit noch noait meimakke en ik bin wat draaierich, it spint my allegear in bytsje. Ek as ik opstean, tink ik no, giet it te snel.
Is der by jo, ha jo ek as jo nei de wc te gean, rûke jo dan ek wat? Is dat in wat swietere geur dan normaal?

Oh, de smaak is dus ek frijwol folslein fuort.
Ja, it is net hiel fijn wat ik allegear drink, mar ja, dat is ek it iennige wat ik dan drink.
Wat drinke jo noch mear neist de sinas?

No ja, dat lest de dorst in bytsje ha ik it idee, ik ha limonade ek wol probearre hear, dat is ek wol yn 'e hûs, allinnich ja, nee, it is net hiel, it komt net hiel fijn oer.
Uh, dat is nuver, en uh, dy pine yn 'e foet, hoe is dy pine dy't dêr sit? Is dat in dof, hast ek in dof gefoel yn 'e teannen?
Ja, it is inderdaad, se hingje deroan en it kloppet in bytsje, mar dat is it dan ek. Ja.

Want uh, dan kinne we even sjen, wat ik op dit stuit, wat ik allegear no hear, is dat it mooglik wêze kin dat jo uh, diabetes ha.
Oh, dat bart my wol iennige soargen hear. Diabetes.

Ja, jo binne ek al aardich op leeftiid, yn 'e, achter de sechstich. En it kin hiel faak komme dat wy, wannear't jo op leeftiid komme, dat uh it lichem wat minder giet wurkjen, en dan kinst uh, diabetes krije. Want jo hienen dêrfoar noait ergens lêst fan? Altyd gewoan alles gewoan goed trochgien?
Helemaal niks, mar dit giet toch wol gewoan oer? Ik hoech toch mar gewoan even yts oan te passen en dan is it toch oer?
It is inderdaad in lytse oanpassing, inderdaad op dieet, dat kin al hiel folle dwaan. Want it kin wêze, want diabetes type twa, wannear't dat, it kin, en we binne der moai op tiid by, dan kin it wêze dat jo net hoege, gjin pillen hoege te slikken en gjin ynsuline hoege by te spuitsjen.

No, it is mar krekt wat der yn 'e oanbieding is eigentlik.
Ik soe it sawiesa, even sjen dat we dan fan de sinas ôfgean. En dat we dan of nei zero-dranken gean, dus wêr't gjin echte sûkers yn sitte, mar gewoan, ja. En by de tee, dogge jo ek sûker yn 'e tee?
Nee, absolút net, oars is it net te drinken.
Oké, dan is dat wol goed. En dan sille we fanút dêr even fierder sjen oft we dat al wat oanpasse kinne, as we de sûkers der even úthelje, oft jo jo dan alwer better fiele.
Oké. En wat mear? Stel no, dat ik dit ha, dit hiele gekke diabetes twa, ha jo it oer? Oké, wat, wêr kin ik wat fine oer dizze sykte? Wat is dit? Wêr ynformaasje?
Yn 'e wachtkeamer pamfletten lizze wêr't ynformaasje op stiet, mar ik sil ek mei jo no fierder gean, hoe't it presys yn syn wurk giet. Wannear't uh, yn, wannear'tst ytst, dan krije jo, dan komme der sûkers yn it lichem, allinnich dy sûkers, dy, dat is yn de foarm fan glukoaze hjit dat. Dat sit yn it bloed, mar dat, uh, wolle wy opslaan, sadat wy, wannear'tst ytst, datst dan even in reserve hast en dat wurdt dan in Mar. Mar wat faak ek it gefal is wannear't jo op leeftiid binne, uh, wurdt it lichem wat ûngefoeliger dêrfoar. Dus dan slagget it lichem net mear helemaal goed om dy sûkers om te setten yn de reservebrânstof. Dus dêrtroch bliuwe dy yn it bloed sitten en dat is net hiel goed foar it lichem. Dat is ek de reden fan wêr't jo wat minder, it sicht wurdt wat minder. Dat uh, wat jo al fertelden, dat kin dêr ynfloed op ha.
Oké. Wat in gekke sykte eigentlik.
No ja, it is, ja, it wurdt, froeger waard it ouderdomsdiabetes neamd omdat it, ja, it lichem is al hieltyd oan 'e gong en it is gewoan wat ûngefoeliger dêrfoar wurden. En in hiele goede remedy dêrfoar is, is de sûkers te ferminderjen. Sadat uh, überhaupt der minder sûker yn it systeem, yn it systeem sels sit en uh, dat it uh, lichem net fierder ûngefoeliger derfoar rekket. Want it begjint in bytsje, it kin de sûkers net mear omsette en dat giet dan fierder nei uh, wêr't, omdat je dan dus konstant te folle sûkers binnenkrije, wurdt it lichem in bytsje, wurdt it in bytsje, wurdt it lichem ûngefoelich foar de ynsuline dy't jo oanmeitsje.

Nee, wat it, wat dat júst docht, dat is it lichem ek wat ekstra's even in boost te jaan, om derfoar te soargjen dat de sûkers wol wer kinne.
Oké. It klinkt in hiel frjemd yts allegear, mar goed, wat kin ik der mear oan dwaan dan?
Uh, no ja, sawiesa bliuwe bewegen, aktyf te bliuwen, dat is überhaupt yts wat gewoan even goed is foar it lichem yn it algemien. En it foarnaamste is eigentlik de sûkers wat te ferminderjen. Dat is ien fan de grutste dingen dy't we dwaan kinne dêrfoar.

Sjoch it net as in dieet, it is mear dingen ferfange. Yn stee fan de sinas mei sûker, datst de sinas sûnder sûker, mei de nepsûker drinkst.
Oké, oké. En wat noch mear dan? Ik bedoel, hè? Ja, ik snap it net helemaal hear, mar wat moat ik der noch mear, wat kin ik der noch mear oan dwaan dan allinnich gjin sûkers? Ik bedoel, ik ha it ek al net yn 'e tee.

Ik bedoel, de sjem dy't ik op 'e bôle ha, dat kin ik toch noch wol brûke?
Nee, sjem dat is letterlik sûker eigentlik. Dus ja, do kinst noch wol sjem ite, mar dat is dus ek wer gjin de sjem mei dan minder sûker.

Ja, se stean faak neist elkoar yn it skap, dus it is, it binne hiele lytse oanpassingen dy'tst dwaan kinst.

It is mear, ja, it is ferfange.
Mar ik kom der wol ôf, hé, ik bedoel ja, ik bin miskien âld, mar ik bin ek noch net ûnder de grûn.
It kin, we binne der no moai op tiid by, dan is it mooglik dat it inderdaad net nedich is om te spuitsjen of piltsjes te slikken, allinnich dat betsjut wol dat der echt dieetoanpassingen komme moatte.

We kinne fia, wy kinne fia de húsarts kinne wy trochferwize nei in diëtiste, dan kin, dan kin, dy kin dan in dieet op maat meitsje fan wat noch wol sa min mooglik ôfwykt fan wat it eartiids wie nei in wat nijer.

No, moai om te hearren dat jo der gelyk goed yn stean om gelyk oan de slach te gean. Dan gean wy in ôfspraak meitsje by, by in diëtiste en dan sille we, en dan sille we dan iens yn 'e safolle tiid sille we even foar sûker prikke, fan bliuwe de sûkers normaal yn it lichem. En dat is in hiel lyts prikje, dat is gewoan yn 'e finger en dan uh, kinne wy mei in apparaatsje mjitte fan hoefolle deryn sit.
Oh, dat hoech ik dus net sels elke dei te dwaan no.
Nee, dat is, ja, dat is wol yts wat daagliks moat.
Oh, toch wol, oh jee.

Moat ik elke dei dan weromkomme?
Nee, net elke dei. We sille it trochnimme en dan útlizze fan hoe't it apparaat wurket, en dan kinne jo it allegear selsstannich dwaan, dan hoege jo net, dat kinne jo lekker thús op de bank dwaan.
Mar dêr sit natuerlik ek wol wer in wachttiid achter.
Uh, dat falt bêst wol ta. Dat kin gewoan by de húsarts, kinne wy dat útlizze.
Oké.
En ja, dan moatte we gewoan even in ôfspraak meitsje dêr.
No ja, vooruit dan mar.
Ha jo ek noch oare fragen?
Nee, litte we mar metien dy ôfspraak meitsje en prikke.